Ik bin belle troch jo húsarts en dy woe dat ik ris even by jo kaam sjen want ik begriep dat jo wat klachten hienen by de heup.
Ja, kloppet. Ik ha al in tiidsje lêst fan 'e heup. Pine. En it is geregeld wat stiif. En dy pine dy sit it measte yn de lies, dus oan de binnenkant, hjir. En it straalt ek wol út nei beneden, sels nei de knibbel ta.
En wat binne de mominten op de dei dat jo der it meast lêst fan ha?
Uh, no moarns. As ik krekt út bêd kom. Dan is it echt wol stiif en dan duorret it ek wol even foardat ik wat op gong bin en de heup wer goed kin bewege. En, ja ek as ik in skoft stilsitten ha dan ha ik der lêst fan.
Dus ik begryp dat op it momint dat jo in tiid dy rêst en op it momint dat jo wer yn beweging komme dat dan de measte lêst is.
Ja, dan ha ik de measte klachten.
En at jo yn beweging binne, fiele je dan ek pine?
Ja, ek dan ha ik wol pine, mar minder dan wannear't ik ynaktyf west bin.
Ja. En watfoar aktiviteiten, of wannear belemmert it jo it meast?
Ja, at ik in flink stik moat rinne. Dan, ja, dat lukt net goed mear.
Hawwe jo it ek bijvoorbeeld by, at jo sa troch de dei hinne sjogge wat jo thús dogge, wat jo bûten dogge, wat binne dan de aktiviteiten wêrfan't jo sizze, dêr ha ik no dan echt wol muoite mei?
Uh, yn 'e tún beuzich, dêr ha ik muoite mei. Treprinne is lestich, skjinmeitsje is lestich. Ja, dus de aktiviteiten dy't, ja ynspanning freegje, ek wêr't de heup by betrokken is.
Ja. En hoelang ha jo de klachten al?
Uh, ja lestich te sizzen want it begûn natuerlik mei in bytsje pine en geandewei waard it erger. Al mei al tink ik, no in maand of fiif?
Ja, presys. Binne jo der ek al mei nei de húsarts ta west?
Uh, nee dat noch net.

Ja, at it hiel pynlik is dan nim ik wolris wat paracetamol mar dat, ja dat mei eiglik gjin namme hawwe.
Nee, presys.
Ik ha der gjin medisinen foar foarskreaun krigen.
Binne jo oer it algemeen iemand dy't in protte yn beweging is? Binne jo in aktyf persoan? Of binne je wat rêstiger oer de dei hinne?
Ja, ik bin wol in aktyf persoan. Dêrom sit it my ek sa yn de wei.
Ja, it soe kinne dat it heupslitaazje is. Artrose. Mar dat is yts wêr't de húsarts jo mear oer soe kinne fertelle en ek om te sjen watfoar medisinen oft dêr goed by soene kinne passe. Hawwe jo ek alris neitocht oer it ynskeakeljen fan in fysioterapeut?

No, dat hat ferskillende oarsaken. Je kinne tinke oan dat hoe âlder je wurde, hoe minder oft de gewrichten wurde, dus de leeftiid spilet dêr seker yn mei. It kin ek wêze dat je, dat it fanút oerbelêsting komme, dus dat jo sa aktyf binne wêrtroch't de boel oerbelêste wurdt. En soms spilet it gewicht ek mei, mar dat sjoch ik dat dat by jo net oan de orde is.
Nee, dat tink ik ek net.

Uh, nee net dat ik my kin herinnerje dat ik oait earder lêst hân haw. En it is op dit momint ek foaral oan de rjochterkant, en ik wol eiglik sjen te foarkommen dat it ek oan de linkerkant ûntstiet.
Dat snap ik.

No, dat hoecht net. Dat hinget ek ôf fan hoe't jo, hoe't jo bonken, yn watfoar steat oft se binne en hoe't de spieren dêromhinne belêste wurde of net. It kin wol wêze omdat je no de iene kant pine hawwe, dat je de oare kant mear brûke, dus dat dy mear belêste wurde wêrtroch't dêr ek wol slitaazje soe kinne ûntstean. It is belangryk om wol te sjen fan, yn hoefiere belemmert dit jo op in dei en soene je dêr ris nei de húsarts ta moatte om te sjen dat jo in trochferwizing soene kinne krije rjochting de orthopeed. En in orthopeed kin mei jo sjen fan, is de slitaazje sa slim dat je wellicht yn oanmerking soenen kinne komme foar in keunstheup.

No, op dat momint kinne je, it kin derfoar soargje dat je minder pine hawwe. Dat is natuerlik altyd it doel mei in keunstheup. Dus dat de pine fuortgiet, dat jo wer better mobyl binne. En op it momint dat jo better mobyl binne kin ik my ek sa foarstelle dat jo kwaliteit fan leven oars derútsjocht dan dat it no docht. Want ik hear jo wol sizzen dat it in protte fan jo freget gedurende de dei yn de aktiviteiten dy't je toch graach wolle dwaan.
En, mar at we it dan oer in keunstheup ha, dan wurdt nim ik oan de hiele heup ferfongen, net allinnich it rjochterdiel wêr't ik lêst fan ha.
No, der kinne onderdelen fan de heup kinne ferfongen wurde, de kop of de kom, of der kin. Dus it is mar krekt wêr't de slitaazje presys sit en de orthopeed dy bepaalt dat. Dus wêr't it begjint is by de húsarts, dy kin jo trochferwize nei in orthopeed, en dy besjocht wat is der presys oan de hân. En op it momint dat dy dat fêststeld hat, dan jout dy in plan mei fan sa sjocht it derút foar jo, dit is it bêste, de bêste mooglikheden. En vervolgens biedt it sikehûs ek voorlichtingsbijeenkomsten oan wêr't jo troch de hiele operaasje meinaam wurde. En jo komme vervolgens op in wachtlist tot de operaasje plak kin fine.
No, dúdlik. En yn de tuskentiid, is it dan ek mooglik dat ik medisinen krij tsjin de pine?
No, dat is yn oerlis altyd mei de húsarts natuerlik. Wat jo wol al dogge is om paracetamol te nimmen, dat kin seker ûndersteune om it yts draachliker te meitsjen oer de dei hinne. En wat je ek soenen kinne overwege is om bijvoorbeeld ibuprofen te nimmen, dus ûntstekkingsremmers. Dat helpt soms ek wol. Dat is soms even sykje nei de
No dúdlik, dan sil ik in ôfspraak meitsje mei de húsarts om my te litte trochferwizen nei de orthopeed en dan sil ik oanjaan dat ik graach, ja pynstilling soe wolle.
Ja. Moatte we noch even troch?

Noch even terugkommend op hoe't de pine jo beperkt, ik ha noch wol wat fragen hear. Oer hoe't de pine jo kin oer jo dei. Hoe sjocht jo nacht derút, hoe is jo nachtrêst?
Uh, no ik gean meastal rûn in oere as tsien nei boven. En foarhinne foel ik altyd wol rûn in oere as healwei alven yn sliep, mar tsjintwurdich lukt dat steeds lestiger omdat ik, ja seker at ik gean lizzen dan ha ik echt wol in bulte pine. En seker at ik draai of lis te woelen. Dan, ja dan ha ik echt lêst fan de heup wêrtroch't ik, ja net al te bêst sliep.

Ja. Hawwe jo al yts probearre om better te kinne sliepe? Wat binne dingen dy't jo al probearre ha?
Ja, ik probearje dan altyd meditaasje-oefeningen te dwaan. Bodyscan, sadat ik myn rêst behâld en net frustrearre reitsje oer dat ik wekker lis. Ja, kopke tee. Gleske molke. Mar fierder net.
Nee. En jo brûkten sa no en dan paracetamol, seine je earder al. Wannear brûke je dat? Of hoe faak, of hoefolle?
Ja at ik wit dat ik aktyf sil wêze en ik wit dat ik lêst fan de heup krij, dan nim ik foarôf paracetamol.
Nimme jo dat ek foar de nacht?
Nee, dat noch net.
Dat soe wellicht in idee wêze foar jo. Om in spegel op te bouwen oer de dei, ek in goed wurd. Sadat jo je aktiviteiten wat better yn balâns hawwe mei de paracetamol. En dat soe ek kinne helpe yn 'e nacht.
Ja, goed idee. Dan sil ik dêr ek mei begjinne.

Binne der dingen wêr't jo tsjinop sjogge? At je sa'n operaasje moatte ûndergean?
Ja, seker wol. It liket my behoarlik yngripend.

Ja, ik tink dat ik, ik soe wol opsjen tsjin de operaasje op sich. En ik gean der ek fan út dat der noch wol in aardige perioade fan refalidaasje achterwei komt.
Ja. Want dat is inderdaad nei de operaasje, dan fynt der in refalidaasjemomint plak. Mei begelieding fan in fysioterapeut en dêrmei bouwe je geleidelijk oan jo aktiviteiten wer op. Mei natuerlik as doel dat jo wer minder pine hawwe en better mobyl binne.
En kinne jo ynskatte hoelang't ik dan ûngefear út de running soe wêze?
No, dat hinget ôf fan jo fitheid op dat momint, foar de operaasje, en dat is wol wat persoansôfhinklik. Mar soms is dat mei in pear wiken. En sommige minsken wurde opnaam foar in refalidaasje. En binne dan in perioade yn in refalidaasjesintrum. En sommige minsken kinne dat ek thús. Der binne wol risiko's, by in operaasje. Dan moatte je tinke oan dat der ynfeksje kin ûntstean. Dat de keunstheup wer los kin litte. En dat binne komplikaasjes dy't de orthopeed mei jo ek trochsprekt. Fan hoe faak oft dat foarkomt, en hoe't je dat ek it bêste kinne foarkomme.

Ja. At jo sjogge nei stel dit soe de útkomst wêze, dat jo operearre wurde, watfoar minsken of watfoar netwurk hawwe jo om jo hinne foar steun of foar help dy't jo kinne helpe tidens de perioade thús at jo beperkt binne, nei de operaasje yn it herstel?
No, myn man is mei pensjoen, dus dy kin my wol bystean. Us dochter wennet yn de buert dus dy soe ek wol yts foar ús kinne betekenje.

Uh, ja ik werk sels noch dus ik, dan soene we wol moatte sjen hoelang't ik útskeakele bin en net oan it wurk kin.
Ja. Okee, no folgens my hawwe we al hiel wat by it ein hân. Binne der noch fragen dy't jo hawwe of dingen dy't jo troch de holle spylje?
Nee. Ik tink dat we it measte wol besprutsen hawwe en dat myn earste stap is om nei de húsarts te gean.